Zo. Do komst muoilik binnen rinnen.
Ja. Ja, ik ha dus echt sûnt fan 'e moarn, ha ik echt pinebúk en ja, dat is echt wol, wol hiel heftich, hear.

Ja, it sit in bytsje, ja, ûnderyn, bytsje rjochts en ik fyn it wol, ik ha dit noch nea echt earder hân ofsa, dus ik fûn it wol echt nuver. Ek wolris in bytsje om de nâle hinne, fiel ik it soms. Dus ja.
Oké. Want is it ek sis mar datst seist fan goh, it is wat rûn myn navel begûn en vervolgens wat ôfsakke nei dy ûnderbúk?
Ja, no't jo dat sa sizze, tink ik dat wol, ja. Dat dat wol sa is.

En it is sinds fan 'e moarn?
Ja, en ik ha dus ek twa kear oerjûn, sûnt fan 'e moarn.

Ja, nee, dat is wol, ja, dat, ja, en ik ha dus wol noch besocht om wat te iten, mar dat kaam der ek wer.
Dat kaam der ek wer út.

Oh jee. En hast noch wol wat drinken hân?
Ja, ik ha wol in bytsje wetter hân. Dat, dat, ja, dat bleau wol in bytsje binnen, mar fierder ha ik echt gjin sin oan iten mear no.
Nee, dat snap ik. En hast hjoed noch poept?
Ja, ik hie dus ek wol lêst fan diarree, dochs wol. En ik ha wol, no ja, foardat ik hjir kaam, ha ik noch in diarreeremmer nommen, omdat it wol heftich wie ek.

Dus goed. Dus as ik it goed begryp, dan hast sinds fan 'e moarn pinebúk. It is wat begûn mei rûn de navel, it is stadichoan wat nei beneden sakke en do hast twa kear spuid en do hast ek diarree hân.

Ja. Ja, dy kaam út op achtentritich komme ien graad, dus dochs ek wol koarts.

Nee, nee, want ik wit dit net echt, wat dit no wêze kin, want ik ha dit dus noch nea earder hân, ek noch nea earder heard, want ja, nee.
Nee. En do hiest noch net even oan ChatGPT frege wat it wie?

Uh, hé, hoe bist hjir kaam?
No, ik bin hjir wol mei de auto kaam.
En hast sels riden? Ja. En hoefolle drompels binne der ûnderweis fan dyn hûs hjirhinne?

Dus dat is gelokkich.
Hoe wie dat?
Dat foel gelokkich ta, want dat wie echt, nee, ik ha dus, ja, hoe dan ek ha ik dus mear pine by it beweegjen en djip sykheljen en no dus, ja, mei dy drompel, dat wie echt hiel ferfelend, ja. Doe moast ik even stopje ek.

Moast echt even wer op adem komme.

Ja, dat wie ynienen wol heftich ja.

Ja. Mar is it dan wol fertroud datst sels autorydst?
No ja, ik bin, ja, ik bin allinnich, dus ik tocht no ja, dat slagget wol. Mar ja.

Och jemig, jong. Hè, wat in toestand.

Uh, ja. Goed, ik wol al even dyn, ik bin wat eigenwiis, dus ik doch sels even in termometer yn it ear, ik wol sels ek even witte wat dyn temperatuer is.

En ik wol dyn búk graach even ûndersykje. Dus dan hoecht, it spul hoecht net hielendal út. It shirt in bytsje omheech, broek in eintsje nei beneden, dan komme we in hiel ein. No ja, dyn temperatuer is inderdaad, hiest no al achtentritich trije.
Oh, it is al omheech gien.

Nee, dat die noch wol ekstra sear.
En toen ik him losliet, wie it noch ferfelender.
Oh ja. Ja, no't jo dat sizze, ja, dat, ja.

Oh. Ja, wat is dat dan?
No, de blindedarm sis mar. Uh, by de oergong fan de tinne darm nei de dikke darm, dêr ha we in wormvormig aanhangsel sitten. Uh, froeger, yn 'e oertiid, hie dat in doel, tsjintwurdich net mear. Uh, en in inkelde kear kin dat ontstoken reitsje.
Ja.
Uh, en ja, tot no ta is de behanneling dêrfan eigentlik dat we dat ding derúthelje.

Mei in operaasje.
Ja, en is dat dan echt nedich. Of, want, ja.
No, dat is, witst, dêr gean ik eigentlik net oer. Ik stjoer minsken dy't dit ha altyd nei it sikehûs.

En dan bepaalt de sjirurch, dy giet mei in echo sjen, dat docht dus ek wer sear want dan drukke se dêr mei echokop op dy búk en dy giet dan sjen, hoe heftich is it en kinne we dit sa gewurde litte en giet it wer oer? Of is it sa ontstoken dat we it operearje moatte?
Ja, dus it soe kinne dat it ek wer oergiet.
Ja, soms dogge se it ek mei antybioatika, dat se sjogge fan hé, kinne we it mei antybioatika tot rêst krije. Mar dat hinget derfan ôf hoe heftich it is, mar as ik sjoch datsto eigentlik net rjochtop rinne kinst, dan tink ik no, dit. Hm. Ik, ik wit it net.

Dus uh, it goede nijs is wol sis mar, froeger dan krigest in snee fan acht sintimeter yn 'e búk, tsjintwurdich giet it mei in kijkoperatie. Dus krijst trije gatsjes yn 'e búk en uh, no, we binne no al middei, dus ik tink datst der ien nachtje bliuwe moatst, mar ik ha wol meimakke dat ik minsken moarns hinne stjoerde en dat se deselde jûns alwer thús wiene mei in blindedarmontsteking.
Oh, dat is ek wol goed, goed nijs ja. En dat is ek ja, sûnt fan 'e moarn, dus ja.
Ja. Dus uh, ik gean even beljen mei it sikehûs. Ik soe wol graach wolle datsto ek even iemand bellest want uh, witst, nei it sikehûs is it wat fierder dan hjirhinne en it liket my net ferstannich datst sels rydst.
Nee, dat, dat moat ik dan mar dwaan, ja.
Ja? Is der iemand dy't mei dy mei kin?
Ja, hear. Dat, dat slagget wol.

Nee oké, dus dan ha ik der dêrnei ek fierder nea mear lêst fan.
Dan bist der foar altyd fanôf.
No, dat is wol goed nijs dan.

Ja. Ja.